No, fertel ris even, hoe giet it mei jo?
No, net sa bêst. Ik bin foarrige wike fallen.

No, drekst nei de, nei de dokter natuerlik. No, heup stikken. Noh, ik ha al, ik ha al sa'n protte lêst fan, dus ik bedoel, ik begjin steeds skever te rinnen. Dus uh, it is net bêst.

Nee. En operearre oan 'e heup? Oan 'e rjochterheup? En no wer thús. Ja. Hoe giet it rinnen?
No, uh.
Jo hoastje nochal. Ha je sin yn in sigaret?
No, wol, wol in bytsje.

Mar ik sit hjir ek, ik wit net oft it foar jo ek net sa hiel noflik is.

Ja, ik moat dat wol probearje fan de arts, mar it docht echt, echt sear hear. Ja.
Hat ek wat tiid nedich, hè.

Om te herstellen fan sa'n operaasje natuerlik.

Ja, en witte je, rinnen is ek wol goed foar it herstel natuerlik, want dan uh, dan uh, dan hast uh, dan bist mobiler, hast wer minder kâns op in tromboaze ofsa. Hè, je binne operearre, dus je ha in skoft op dy operaasjetafel lein.

Dus dan uh, aansten krijst in longemboly of in uh.

In longemboly.

No, dat is in stolsel yn 'e longen, ik wol jo net bang meitsje fierder hear, mar it falt wol mei. Of in, uh, hoe hjit it, mei de foet, in uh, no, kom ik straks op.

Uh, hat de arts ek wat sein oer jo gewicht?
Ja, uh, dat it wat minder wol wêze koe.

Ja. Want it is, is allinnich mar better foar je genêzing, hè.
Ja, dat wit ik ek wol. Ja.
It is wol lêstich natuerlik.
Ja, ja, goed, ja. Ik bin ek uh, ik bin ek al sânensantich, ik ha ek net sa'n sin om no noch op dieet te gean.

Ik bedoel, ik ha myn sigaretsje, myn jeneverke, ik fyn it allegear wol bêst. Ja. Ja, se hoege my neat te fertellen wat ik dwaan moat.
Nee, hè. Nee. Mar ik hie ek begrepen dat jo, want jo binne, faak as je sânensantich plus binne, dan, en je brekke wat, dan wurdt der sjoen fan, dan wurdt der sjoen nei de tichtheid fan je bonken.

Uh, jo binne ek troch in scan west ha ik wol heard.

Ja, dat docht, ja, de dokter dy sei wol yts fan ja, uh, osteoporoaze ofsa hie er it oer. Mar ik snapte net sa goed wat dat no presys wie.
Ja. Dat is, osteoporoaze, dat is uh, as je âlder wurde, sommige minsken ha sneller lêst fan dat hun bonken net ticht binne, mar dat der wat keammerkes, luchtkeammerkes, tusken de bonken binne. Dus de bonken, dy binne wat poreuzer.

En ik sjoch oan jo, jo rinne ek, hè, jo binne wat krom, no ja, jo binne lêsten fallen, dus dat binne allegear dingen dy't sjen litte dat jo gesteldheid fan jo bonken, dat it gewoan net goed is.

Dus dat is, dat is eigentlik bêst wol hiel slim.
Ja. Ja. Oké.
Want as jo no, jo binne sânensantich, dat is hartstikke jong noch.

En jo ha no lêst fan brutsen, jo binne fallen en dan ha jo direkt de heup brutsen. Dus ja, stel je foar dat jo wer falle, en jo brekke in earm of wit ik folle wat, dan binne jo wer fierder fan hûs. It wurdt der net better fan yn alle gefallen.
Nee, nee. Mar is it gefaarlik, osteoporoaze?
No, it is net levensgefaarlik, mar it is net uh, it is net, ja. Ik kin net sizze, ik wol net sizze hoe gefaarlik oft it is, as it echt hiel gefaarlik is, dat wit ik sa ek net presys hear. Mar it is net goed. It is net, uh, wat we wolle. Mei âlde bonken.

Dêrom is it ek goed en hiel belangryk dat jo goed ite, sûn ite, dat jo genôch molke krije, genôch eiwiten krije.

Hè, krije jo wolris in aike? Of krije jo wolris molke of sûpe?
Ja, in gleske sûpe wol, mar uh, ja, sa no en dan in aike, mar froeger mocht it dan ek wer net, want dat wie dan slim foar it golesterol.
Ja, júst, seinen se dan hè, mochtst mar ien aai yn 'e wike ha. En no sizze se, oh, meist elke dei wol in aai ha.

Ja. Júst, ja.

Nee, osteoporoaze is net goed.

Nee.

En dêrtroch, hè, dêrtroch uh, osteoporoaze en fitamine D is ek hiel belangryk, dat hat ek mei osteoporoaze te meitsjen.

Ja, dat soe ik ek wol mear dwaan moatte eigentlik. Ja, ja, de dokter sei al, dy hie ek fitamine, bloed ôfnommen om te sjen nei de fitamines. No, B-tolve wie te leech, uh, fitamine D wie te leech. Dus dat, oké. Moat, dus ik moat mear nei bûten?
Ja, mear nei bûten. Mear rinne.

Ja, mar dit is wol in, witte je, om it, je genêzing better te krijen, om je, dat je wer in fitte sânensantiger wurde, is wol belangryk dat je wol, dat je rinnen bliuwe. En natuerlik hoege je net de triatlon te rinnen of je hoege net de avondvierdaagse te rinnen ofsa.

Mar alle, trije kear deis, even nei de brievebus hinne en werom.

Dat skeelt al.
Dat makket wol út.

No ha jo je betsjinje litten.
Ja, froeger wie dat normaal.
Ja, Ja, froeger wie dat normaal. Mar ja, tsjintwurdich leve we yn in oare tiid, no.
Ja, dit is in, dit is in rare tiid, ja.
En fine jo it ek lêstich? Want jo rinne steeds krommer, hè. Ha jo ek, want jo rinne, ha jo net in stok ofsa?
Uh, nee, ja. Ik ha überhaupt, ik wol sa min mooglik help eigentlik, want uh, ja, goed, ik wol thússoarch, dy leaver ek net. Ik fyn dat allegear mar neat, dat, ik fiel my sa âld dêrtroch, dus sa'n stok fyn ik ek bêst wol in stap, om dêroan te begjinnen.
Hé, en ris nei de sportskoalle ofsa.

Ja, fan dy testosteronbommen, dy.
Nee, mar dan gean jo jûns net, dan gean jo gewoan oerdei. Moarns om tsien oere, is hartstikke gesellich, hast allegear fan dy minsken ek fan jo leeftiid. En dan ha je ek spesjale, kinst nei in groepsles, of yndividueel. En dan kinne se sjen fan hé, wa, wa binne jo, wat ha jo nedich, om dy, want bewege is ek hiel belangryk foar osteoporoaze.

Is hartstikke belangryk.

Spier uh, spier, hoe hjit it, krachttraining, dat dy spieren ûntwikkele wurde.
Swimme, kin dat ek?

Dus dat is, dan soene je op 'e rêch swimme moatte.
Ja, oké. Ja, ja. Ja, ik snap wat jo sizze, mar it, wat foar my no in bytsje de grutte stap is, it docht gewoan allegear sa'n pine. Dus dan kinne jo wol sizze fan ja, jo moatte mear rinne, mar uh, dan wol ik earst wat ha tsjin dy pine, want it is natuerlik net leuk om sa rûn te rinnen.
Nee. En watfoar ha jo, of krije jo al yts tsjin de pine?
Uh, ja, nee, ja. Sa no en dan in jeneverke, dat helpt wol.

Nee, tydlik.

Mar dat mei eigentlik ek net fan de húsarts.

Ja. Trije kear deis?

Ja. Sommige minsken krije fjouwer kear deis twa.
Fjouwer kear deis?
Ja, sommigen meie fjouwer kear deis twa parasetamol. Mar omdat jo, jo binne, jo kinne trije kear deis wol parasetamol nimme hear.
Oké. Mar is it net, want ik, no ja goed, de húsarts dy hat al sein, dat moatte jo eigentlik net kombinearje mei alkohol want dat metabolisearret en dy is hiel slecht foar de lever.
Nee, mar parasetamol kin altyd wol.

Ja, ja. Want moat ik by parasetamol, moat ik dan ek oan de magebeskermers?
Uh, nee. Ha jo no lêst fan 'e mage?
Ja, ja. Ja, in bytsje. Ik ha ek noch gjin moarnsiten hân.

Ja, goed ite moarns.
Parasetamol, dat is ek, ha jo net wat sterkers foar my? Ik bedoel.
Ja, nee. Nee, de parasetamol is altyd de standert, dêr begjinst mei. Trije kear deis parasetamol.

Brûk dat earst foar in pear dagen, dan sjogge we dan fierder.

As dat net helpt, dan kinne we altyd sjen fan hé, wat kinne je mear ha.
Ik sil, ik sil noch, yn 'e krante lês ik altyd fan it wurdt steeds makliker makke om uh, om uh, om opioïden ensa te krijen en uh, en dan wurdt my hjir no ferteld dat ik oan 'e parasetamol moat.
Ja. En sjoch, jo binne thúskaam mei dy oxicodon fan it sikehûs.
Ja, dat wie moai, ja.
Ja, dat wie moai. Mar it is hartstikke goed dat je dêrmei ôfboud binne, want je ha dy snelwerkende en je ha dy koartwerkende oxicodon ha jo hân. Ja, ja. En dit binne je moai fan ôf, dat ha je in moai ôfbouskema ha jo hân fan dy oxicodon. No, en no gean we gewoan wer fierder, oer op de parasetamol. Mar dy hiene je tidens dy oxicodon, hienen je dy parasetamol ek al hân eigentlik. Hè, dy brûke je altyd al.
Ja, presys, ja. Oké.
No ja, en soms hast inderdaad fentanylpleisters. Dy kinne ek plakt wurde.
Oké.

Ja, oké.

Dat is tsjin tromboaze. Ja. It wie in soart, ja, antytromboazeprikken.
Wat docht sokyts dan?
No, dat foarkomt dat jo tromboaze krije tidens de, omdat je tidens de operaasje stillizze, ha je mear kâns op tromboaze.

Tromboaze yn 'e, yn 'e.
Dat is in bloedprop, toch?
Ja, in bloedpropke yn 'e fuotten of yn 'e longen of yn 'e holle, yn 'e harsens. Of by it hert. En dêrtroch krijst, krijst dy, dy fraxiparine krijst dan. In prik. Mar dy ha je yn it sikehûs ha je dy hân, dus dêr binne jo no, binne jo dermei opholden.
Bytsje sa as, as de goatstien ferstoppe sit, fan dat spul
Ja, júst, sayts.
Ja. En dat, mar dat osteoporoaze, is dat, kinne myn bern dat letter ek krije?
No, nee. It is net erflik ofsa, dat net. Nee.

Want osteoporoaze is soms ek wol fan ast in hiel slechte voedingstoestand hast. Asto uh, asto, sjoch, of do hast gewoan froeger altyd te min iten fan alderhande fiedingsstoffen fan iten, hè, gjin molke of gjin tsiis of gjin nuten. Of earten, linzen. Ja, dat koenen we froeger net hè, reade linzen. Mar dat is tsjinwurdich helemaal, helemaal hip.
Ja, fan dat Yndiaaske spul.
Ja, júst, fan dat. Mar uh, dus dat, sjoch as je dêr, dat is is hiel belangryk. As je sokke fiedingsstoffen krije. En sommige minsken krije wol dy fiedingsstoffen, mar dy ha wat mei de mage. Dat de mage bepaalde dingen net goed opnaam, opnimme kin, of dy ha wat mei de darmen. Dat dy net goed, hè, fiedingsstoffen opnimme kinne. Dus dy kinne dan ek osteoporoaze krije.
Want wat dan? Ik bedoel, ik ha wolris sa no en dan lêst fan 'e mage.
Ja, mar je moatte net fan alles betinke.

Wat dan?
Ik ha ek wolris lêst fan 'e mage.
Ja, mar ik bin no wol in bytsje senuweftich dat jo dat sa sizze.

Oké. Dus ik kin noch wol gewoan myn, myn bôle ite en, oké.

En hoefolle roke jo?

No ja, dat is wol in goede stimulâns om minder te roken.
Ja, ja. Se pakke alles ôf. De, uh, ik, ja, ik kin net mear nei de grins mei Dútslân, dat giet net mear mei dy heup. Mar ja, toch wol in pakje sjek per dei.

Is dat, is dat slim?
No, dat is net echt hiel handich.
Oké.

Ja, witte je, it is je eigen keuze as je roke wolle.

Dus ja. As je sizze fan ik bin hartstikke bliid mei ien pakje deis, no, dan soe ik sizze, it is jo eigen keuze.

Mar ik soe it net, ik soe it net, net oanbiede om uh, ik soe net sizze fan hartstikke goed, altyd trochgean mei dy rommel. Ik sil, myn taak is om altyd te sizzen fan miskien kinne jo minder.
Mar is dat dan om, want ik hear ek wolris, ik hie in maat, dy is frij jong stoarn, mar dy uh, dy dronk hiel folle alkohol en dy is yn ien kear stoppe en toen hat dy in kear in insult hân ofsa. Is dat mei roke ek sa? As ik sa stopje soe, dat ik dan sa'n?
Dat je sa'n insult krije?

Noh, ik kin it hast net foarstelle.

Ja. Mar.
En witst, mei osteoporoaze, uh, ja, hè, stel je foar dat je sizze fan goh, ik, uh, soe ik aansten, ik bin bang om nei in fersoargingshûs te gean ofsa.
Ja, dat wol ik net.

Ja, noch krommer. Dat je in hiele dikke bulte op 'e rêch, dat je oan it kwartsjesykjen binne op 'e grûn. Ja, serieus, dat mien ik.
Is dat in medyske term?
Ja, nee, ja. Mar it is gewoan Jip en Janneke.

Oké. Mar ik kin dus wol gewoan sels noch thúswenjen bliuwe.

Mar bewege is belangryk. Hè, fysioterapy. Miskien fysioterapy, dat dy wol oefeningen jaan kin.
Ja, want ja, jo ha it wol oer mear bewege, mar hoe moat ik dat op myn leeftiid noch dwaan?
No, wat dogge jo no foar bewege? Ha je in hûntsje? Dat je dy útlitte?
Nee. Ja, ik rin fan bêd nei de bank en fan de bank nei de wc.
Oh ja.

Ja, hartstikke goed. En wêr is de brievebus?
Uh, it is mar in lyts appartemintsje, dus trije meter fierderop.

Oh ja, op de begane grond. Mar ja, je soenen derfoar kieze kinne om te sizzen fan no, ik gean uh, ik gean alle dagen gean ik even nei it hoekje ta.

Nei de pomp ofsa, of nei de winkel. Ek al ha je net in boadskipke, sommige minsken betinke júst in boadskipke, dat se tinke oh, hjoed gean ik even nei de brievebus en moarn wol ik even nei de bakker. En oermoarn gean ik even nei de slachter of ik gean even by de berne-opfang sjen.
Noch foar sa'n lyts eintsje, dat makket al út?

Mar dat is miskien hûndert, twahûndert meter per dei.
Ja, as je dat in pear kear deis dogge. Dat skeelt al. Dat is altyd better dan helemaal niks.

En in fysioterapeut, dêr hienen we it krekt oer, dy kin ek sizze fan oh, jo kinne bepaalde oefeningen dwaan. Gean mar ris oefeningen dy't jo op 'e stoel dwaan kinne, of oefeningen dy't jo by it oanrjocht dwaan kinne. Uh, of oefeningen mei jo frou ofsa. Dat kin ek wol hiel gesellich wêze.
Ja. Oké. Dus dan moat ik mei dy, hoe hjit dy frou fan de telefyzje, dy Olga?
Ja, Olga, ja. Mar ha jo dat wol sjoen?
Ja, no myn frou dy docht dat wol, mar ik, ik sit dernei te sjen, it sjocht der sa raar út.
Nee, dat is hartstikke leuk. Bepaalde oefeningen. Ha se no noch steeds oefeningen datst op in stoel sitst? Of dat net?

Ja, no ja, begjin dêr earst ris mei. Samen mei jo frou, gesellich. Moarns om tsien oere, dan, dan, dan smakket it bakje kofje om healwei âlven ek wer folle lekkerder.
Ja, ja, dat is wol sa, ja. Kin ik miskien ek in ekstra koekje der noch by dwaan.

Uh.
En dy operaasje, hoe gie dat? Hoe wie it dêr, by dy susters? Yn it sikehûs?
Ja, op sich, it gie wol bêst, allinnich ja, de dokter sei wol fan uh, kinst wol sjen uh, dat jo net al te gesûn leefd ha al dy tiid.
En wat die dat mei jo?
No ja, goed. Ja, witst it sels ek wol. Mar it is net leuk om te hearren.
Mar toch. As de dokter dat dan tsjin dy seit.
Nee, presys. Ja. No ja, de suster dy sei it al, sei it al jierren en myn frou ek, mar.

En jo binne ek wol in bytsje bleekjes. Dat ik tink fan oh, as jo dan bûten binne, dan krije je ek wer wat mear kleur op 'e wangen.
Ja, dat seinen se ek inderdaad. Ja, dy fitamine D, dat uh, dat skynt troch de sinne te kommen ek ensa. Ja. Ja. En kwa fieding, moat ik fierder aaien en molke? Mar?

Hâlde jo fan tsiis?
Jawol. Ja.
Watfoar soarten?
Alde tsiis, Riperkrite. Uh, Bleu-de-Wolvega.
Bleu-de-Wolvega?

Ha ik lêsten yn in restaurant hân, is wol lekker.

Ik bin net sa'n.
Oké, ja. Mar gjin fisk ensa? En dat soart?
Ja, júst, dat is ek wol hartstikke gesûn. Want fisk is ek wol uh, kin ek meager wêze, mar ja, dan moatte je net de fetste fisk nimme, want dan uh.
Nee? Moatst dan júst uh, is it dan?

Omega trije ensa.

Ja, oké. Ja. Ja, oké. Uh, mar, ja, jo ha it krekt wol sein, wat osteoporoaze no allegear is, in bytsje as dat dyn bonken in bros binne ofsa.

Uh, no, trochdatst, ik soe it eigentlik net presys witte, mar folgens my ek trochdatsto gewoan slechte fieding hân hast.

Of omdatsto…

Nee, it komt net troch it roken.

Nee. Mar wol troch it drinken, want it drinken soarget der wol foar dat de mage, dat dy ik fersin ek mar wat.

Oké. Ja. Mar dus.

Mar dus as ik bijvoorbeeld in laktoaze-yntolerânsje ha, dêr kin it ek troch komme? Of gluten?
Glutenyntolerânsje? Ja.

Ja. Oké.
Mar kinst ek wol, hast ek wol havermolke ofsa? Of wat is dat?

Ja. Mar sjoch, dat kinst ek wol gewoan drinke.
Dat helpt ek?

Asto seist, ja, ja. Dat miende ik.

Ja, ik wit net, ik ha, ik ha lêsten op Keuringdienst van Waarden sjoen dat it gewoan, dat se gewoan havermout uh, yn 'e blender goaie mei wat spul dertrochhinne en dan ferkeapje se it my foar trije euro per pakje. Dat is toch net normaal.
Ja, kinst better sels meitsje.

No, as jo dat no dogge. Dan steane je ek noch lekker yn 'e keuken te kokkerellen.
Ja, ha ik ek in reden om nei de, nei de winkel te gean.

Ja. Mar en, mar kin, wurdt it ek noch better as ik, as ik, stel, stel ik hâld op mei roken en ik stopje mei drinken, ik fal ôf en ik yt elke dei in aike en wat tsiis?
Ja, no dan wurde je wer in jongkeardel.

Oké. Mar dat follet dan wer op ofsa, dy gatten.
Ja, dy, der kin fan alles ferbettere wurde. Sjochst ek wol foar âldere minsken, eigentlik asto fyftich plus bist. Dan moatst eigentlik al fitamine D nimme.

Ekstra, hè, neist dyn gewoane molke en wit ik folle watfoar boel dat je al ite. Moatst in ekstra pil fitamine D nimme.

Gewoan by de Kruidvat of wit ik folle wat spesjale. En sjochst ek wol op 'e, op 'e, op minsken dy't âlder binne, sechstich plus ofsa, dat dy ien kear yn 'e wike ien of oar tablet krije tsjin de botontkalking of tsjin de fuotten, foar de bonken.

Dy pil moatte se dan ynnimme op nuchtere mage, moatte se dy ynnimme, moatte se in healoere sitten bliuwe.
Ja, no, dat kin ik wol.
It is wol in bytsje. Jo kinne wol rjochtop sitten bliuwe.

Ja, jo falle net sa maklik om.

Dus dêrom moatst rjochtop sitten bliuwe.

Ja, tongersdei is de pil foar de fitamine D.

Ja, wit ik it. Dat hat sa'n apoteek betocht.

Ja, mar dat is wol, dat sjochst ek faak by âldere minsken, dan ha se in, ien kear yn 'e wike in tablet foar de, foar de osteoporoaze.

En stel je foar, as it net, minsken dy't, krekt as by jo, ja, jo ha dy heup brutsen, natuerlik, dus dan begjinne se faak mei, dan begjinne se faak mei pipetsjes. Om dy op te drinken, elke dei ientsje.

En dan letter kinst ynjeksjes krije, yn 'e búk of yn 'e, yn 'e foet.

En dat is dan ien kear yn it healjier, in ynjeksje yn it liif.
Oh, no, dat is net sa faak.
En dat uh, miskien kinne je dat ris sels dwaan of moat de thússoarch dwaan, dat soe ek kinne. En dat is ek om de osteoporoaze, ja, dat je bonken wer wat better wurde.

Ja, want ik bin no net sa stabyl mear.

As ik no wer fal, dan.
Binne je ek dwyl? As je rinne? Of uh?
As ik sa stean gean, dan moat ik my soms wol even fêstpakke oan 'e tafel, ja.

Ja. Raar yn 'e holle? Sjogge je dan ek dûbeld?

Kin ek mei kin ek mei jo bloeddruk miskien te meitsjen hawwe.
Ja, ja. Ik, ik krij wol bloedverdunners en uh, bêtablokkers ensa, hat dat der ek, kin dat?
Dat soe bêst kinne.
Ja, oké. Ja. En foar de, foar de, hoe hjit dat, druk op de eachkas?
Druk op de eachkas?
Ja, hoe hjit dat? Uh.

Nee, nee. Hoe hjit it no? Ik wit it.
Ik sjoch jo no ynteressant dwaan.

Ja, jammer.
Ja, jammer, jammer. Spitich, ja. Uh, ja, oké. En dy, mar, mar. Oké, stel dat dy parasetamol, it slacht net oan, en ik moat wat swierders.

Ja, dat is wol in goeie fraach.

Ja, dat is, witte je, dan moatte je de húsarts toch even freegje fan wat kin ik dan dêrneist ha? En de apoteek, dy sjocht it ek altyd nei. Stel je voor dat je, je kinne net samar even in diclofenacje of in wit ik wat, uh, ynnimme. Dat moat altyd even yn oerlis mei de apoteek of mei de húsarts.

Dus je moatte net samar even wat by de Kruidvat of by de Etos helje.

Of wit ik it wat der te heljen falt, hè.

Medikaasje tsjin de pine.
Presys.

Ja, benzodiazepines ofsa? Of mei dat ek net tegearre?
No, ik soe it ek net sa, ik soe der wol foarsichtich mei wêze. Ik soe net samar wat, want jo woene dy sliepmedikaasje ha.
Uh, ja, dat.

Oh, dan wolle je it by de buorren stean litte.

En dan wolle je slieptabletten ha.
No, ja, ik wit net, it is allegear net hiel goed natuerlik.
Nee, ja. En in glês waarme molke, in kopke waarme molke, foar it sliepen gean.

Dat is hiel goed. Dat is gesûn foar de, dat is ek hiel gesûn.
Dat binne al lang passearre.
Kopke waarme molke.

Dat is ek hiel goed hear, hiel gesûn.

Froeger hiest noch fan dy blokjes dy'tst dan oplosse koest yn de molke, mar dat mei no net mear.

Dy blokjes, dy bestean net mear.

Oh. Is it dan fan dy langwerpige pûdsjes?
Ja, ja. Mar ik ha dat opsocht, dat is echt wier.

Ja, ja, dy, dy blokjes, dy masjine wie mear as hûndert jier âld en dy, dy wie stikken gien. Ja, it duorre toen ek noch in skoft om noch te meitsjen, dus hast dan dy pûdsjes, ja. Ja. Mar goed, ja. Ik sil der ris nei sjen. Uh, ja. Dus wat, wat is no yn it koart wat jo my oanriede om te dwaan?

Want as je wat minder wege, kinne je ek makliker bewege.

Ja, júst. Ja. En dêrtroch, dus earst it gewicht. Ik kin de diëtiste wol even foar jo belje, dy kin mei jo sjen, net dat je direkt op in hiel strang dieet moatte, mar lytse stapkes, dat is wol genôch. Dat is, dat soe earst al hartstikke moai wêze. Dus earst it gewicht en dan, uh, en bewege. Bewege, eigentlik sizze se, uh, ieder minsk moat yn 'e wike, twa of trije kear yn 'e wike, oh ja, jo binne in sporter fan oarsprong, fan froeger, dus dat witte jo miskien noch wol, mar trije kear yn 'e wike, uh, traine foar it hert.

Datst de spiermassa kweekst. Dat is hartstikke goed foar dyn, uh, foar yn bonken.

En hiel folle minsken tinke oh, ik rin in eintsje, no, ik bin hartstikke goed beuzich, ja, it is wol goed, mar se moatte dêrneist moatte se ek krachttraine, dat se de spieren ek traine.

Wêrom is dat sa belangryk dan?
No, omdat, ja, dat is, se sizze dat dat gewoan hiel belangryk is foar de spieren en foar de bonken.
Ja. Ja, it is in bytsje asof, asofst in tekkentsje om de bonken, uh.

Beskermend kessentsje.
Sjoch, dêrtroch hast minder kâns datst, uh, datst, mochtst falle, datst dan ek wat brekst.

Ja, hiel folle minsken tinke oh, ik fyts alle dagen nei it wurk en dat is wol goed. Ja, dat is ek hartstikke goed, mar dêrneist is kracht ek hiel belangryk.
Dus it is net genôch om allinnich te fytsen of te rinnen.

En miskien kin jo je frou dan ek meinimme yn it geheel.

Want dy is, jo frou is, uh, hartstikke gesellich dan, toch?

Ja, it hoecht foar jo natuerlik ek net.

Nee, dat hoecht ek helemaal net.
Moatst wol in pear foar de gewichtsjes ha.
Mar ik ha ek wolris ien heard, dy sei fan ik gean nei de sportskoalle, mar it is net de sportskoalle, mar dat is myn dagbesteding. Dat is serieus. Dy tocht fan oh, moarns even in bakje kofje. Hiel gesellich. Dus it is ek in sosjaal elemint.

Hat it ek wol.
Ja, dat is wol gesellich natuerlik.
Ja, júst. Dan steane je ek net alle dagen tsjin je frou har gesicht te sjen.
Nee, presys, ja, dat is miskien ek wol leuk, dan ha ik ek wol wat reden om mear nei bûten te gean.

Ja. Oké. Dus mear sporte, mear molke, mear tsiis, mear aaien. En net per se mear pynmedikaasje, behalve parasetamol.
Ja, parasetamol gewoan trije kear deis en net mear. As jo it dêrmei rêde, soe it hartstikke moai wêze.

Ja, wat hechtings sitte der yn.

Uh, lekt wol in bytsje. Ja, wol in bytsje.

En ha se him spiele moatten?

Ja, komt miskien troch it roken.

En as it dan wat pusserich is, dan komt der pus út 'e fizichheid. Dan is it goed om ûnder de dûs even te spielen, dat it skjinmakke wurdt, dat dy troep derút komt.
Ja. Kin ik dat sels gewoan dwaan? Moat dat net mei fan dat sâlte wetter ofsa?
Nee, hoecht net mei sâlt, kin gewoan de dûs. Froeger dienen se de föhn derop.

It drûget der gewoan mei út, toch?
Ja mar, en do hast allegear baktearjen fan bûtenôf dy'tst yn dy wond blaast.

Sa wurde alle, alle kearen wurde, wurde de ideeën wer feroare.
Ja, ja. Presys, ja froeger moast ek noch in sigaar opstekke ast in poppe geboren wie yn it sikehûs.

Mei ek net mear.
Nee. Hé, en dy pleisters dy't je brûke, krije je dy fan 'e, ha je dy by de, by de winkel wei? Of uh? Sit der noch in pleister op 'e wond?
Ja, uh, dy hat de thússoarch uh, of no, nee, dy ha ik by de dokter yn it sikehûs krigen.

Minsken fine it wol lekker, dan fielt it wat beskermd.

Ja, dat der even wat op sit. Ja.
En de foet is ek wat dikker tink ik?

Hè, der sit wat focht. Wat oedeem yn 'e foet. Mar dat heart der allegear by. En sa'n herstel, moatte je wol, wat hat de dokter sein? Hoe lang oft it herstel ûngefear duorret?
Ja. It koe echt wol, koe wol maanden, sei dy.

Mar se seinen wol, moatst eigentlik wol sa gau as it kin, of sels ast tinkst it kin noch net, moatst wer begjinne mei rinnen, want oars duorret it noch langer. Foardatst it witst uh, kinst hielendal net mear stean.
No ja, en de fysioterapeut komt ek altyd wol langs ast oan dyn heup operearre bist. Sjoch, miskien earst ien kear yn 'e, of twa kear yn 'e wike, mar dat rint ek dêrnei wat ôf.
Ja. Oké, no.
En ha jo, as jo dûse, ha jo dan dûsstuoltsje? Of kinne jo stean te dûsen?

Of ha jo dan in dûsstoel?

Mar ik bedoel, ja, it is wol muoilik om oeral by te kommen natuerlik. Mar ik probearje noch wol te stean, ja.

En dan ha jo beugels? Fan de wc? Dat je bijvoorbeeld, as je nei de wc, as jo nei wc ta geane, ha jo dan de wc, is dy wat ferhege?

No, wol slim allegear.

Tocht ik ek. No, tige tank.
No, asjebleaft.